Goeiedei.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
No, ik ha dus lêst fan ja, pine en ja, wurge fuotten en ja, dus benammen by it rinnen eins. En ik tink dat it in bytsje begûn is want ja, twa jier lyn ha ik de foet brutsen en no ja, dat is wol, ik tink dat dat wol goed genêzen is, mar ja, ik ha dêr no wol, dêr dus lêst fan.
Ja. Hé, en welke foet hiest ek alwer stikken hân? Help my even.

Mar do hast no lêst fan beide fuotten?
Uh, ja. Ja. Ja, ik fyn dat ek wol nuver, want it liket oft ja, ja, der siet dan eartiids sa'n holte ûnder ofsa, en it liket wol oft dy no in bytsje ferdwûn is of ja. Ja. En dus, fyn it ek wat, no ja, ik ha der dus ek wat lêst fan by it wurkjen, want ik wurkje dus yn 'e hoareka en dan moat ik lang stean en follle, ja, in soad rinne ensa en uh, ja, dêr ha ik dus dan wol lêst by.

Dus All Stars?

Hast net al te folle steun yn.

Uh, en hoe lang wurkest al yn 'e hoareka?

Twaënhealjier.

Oké. En sinds wannear hast lêst fan 'e fuotten?
Ja, dat is dus sûnt twa jier, want dat is dus begûn.
Nei dy breuk.
Ja, nei dy breuk.

Ja. Goed. Uh, en dêrfoar hiest noait lêst fan 'e fuotten?
Nee, net echt nee. Ja, wolris dan by wat langer stean ofsa, fan in bytsje wurgens, mar ja, no docht it echt sear en no docht it ek wol, soms docht it safolle sear dat ik in parasetamol nimme moat. En dan ha ik ek it idee dat dat noch, no ja, it hellet wol wat út, mar ek net sa'n soad. Dus ja.

Dus en asto seist, ik bin de hiele dei op de fuotten, ja, dan moatte dy de hiele dei dat gewicht.

Ja, en ik wit dat sels ek, dat ik wol wat te swier bin, mar ik, ja, it slagget ek net sa goed om dêr goed wat oan te dwaan, miskien omdat ik ek net echt motivearre bin, omdat ik altyd tocht fan ik ha gjin problemen dêrtroch. Mar as ik no tink fan ja, dy fuotten, dy kinne miskien wol dêrmei te meitsjen hawwe, dan, no ja, dan moat ik dêr miskien mar ris wol wat oan dwaan gean, ja.
No, litte we earst ris even nei de fuotten sjen om te sjen wat der oan 'e hân is en dêrnei in plan meitsje wat we deroan dwaan kinne.
Ja.
Dus. Oh ja, meist earst wolris even de sokken en de skuon útdwaan en de broek in stikje oprolje. En kom mar ris even stean. Oh ja, dan sjogge we inderdaad sis mar dat dy holte, dat dy eigentlik fuort is. Mar dat is by beide fuotten sa. En do hast mar ien foet stikken hân, hè?

Ja, dat fûn ik ek eins ek wol wat nuver.

En dan meist even op 'e bank sitten komme en de fuotten gewoan, gewoan bungelje litte. No, dat is hiel grappich, want do sjochst no, no't de fuotten ôfhingje, dat it boltsje wol, it holtsje wol wer weromkomt.
Oh, ja. Ja, ik sjoch it, ja.

No, dat betekent sis mar dat we soepele platfuotten ha. Uh, no, dat is foar ús in ferskil en uh, yn behanneling ek en yn it ûntstean derfan. Uh, en dy soepele platfuotten, uh, dêr hoege we net safolle mei. As minsken der lêst fan ha, dan kinne we wol wat dwaan om de klachten te ferbetterjen.
Ja, want ik ha der dus wol lêst fan, want no ja, no sit ik dus ek al in wike thús omdat ik dus, no ja.

Gewoan sa wurch wie fan dat wurkjen, want ik merk ek dat, no ja, it kostet wol echt in protte enerzjy ek. En ja, dy pine, dy is gewoan, soms is it echt te folle.

Ja. Dus uh, no, it goede nijs is dat we dit soart soepele platfuotten net hoege te operearjen, of wat dan ek.
Oké. Ja. Oh, want dêr wie ik al wat bang foar, ja.
Ja. Dus dat is net nedich en dus, en uh, de bêste behanneling is eigentlik om dyn fuotten goed te ûndersteunen en dat giet it bêste mei steunsoallen.
Oké, dus dat soe dan helpe?

Dus, en mei steunsoallen, dan bringe we him wer werom. En ja, dyn gewicht spilet hjir fansels wol in rol mei.
Ja, want ik begryp wol wat jo sizze oer dat gewicht, want dat is, ja, dat, dêr ha ik sels noch net echt oer neitocht, mar ja.
Sis mar, gean dizze platfuotten folledich oer ast ôffalst? Nee, dat soe, witst, dat soe ik graach sizze wolle om dy te motivearjen om wat oan it gewicht te dwaan, mar dat soe in leagen wêze. Uh, is it sa dat minsken dy't te swier binne op lettere leeftiid gruttere kâns ha om lêst te krijen fan 'e fuotten, fan 'e knibbels, fan 'e ankels? Absolút.
Ja, want dy knibbels ha ik dus wolris heard, mar de fuotten eins net, dus ja.
Ja, mar ast it betinkst, witst, dy fuotten, dy drage al dat gewicht.

Dus ja, it is net sa gek.
Nee, nee, dat is wol sa, ja. Ja.
As we dit no sa beprate, hè, hast dan sayts fan goh, miskien wurdt it toch tiid dat ik wat oan dat gewicht doch?
Ja, ik tink it wol. Ja, want ik, ik merk it ek wol en ik, ik wit dan net, no ja, ik ha dus wol echt lêst fan dy fuotten en ja, alles wat helpt, wol ik der wol oan dwaan, want ik wol wer gewoan, ja, oan it wurk en ek lang stean kinne, ja.
Ja. Tuurlijk, do bist noch hartstikke jong, dus do moatst noch superlang mei.
No ja, dêrom. Ja.

It siet dy net echt yn it paad.
Nee, en wat jo ek sizze, ik bin ek noch jong en ik ha der noch net echt lêst fan ofsa, dus ik hie der noch net oer neitocht om dêr echt wat mei te dwaan ofsa.

Oké. Hé, uh, en uh, as we it der dan no sa oer ha, hast dan al datst tinkst fan no, hoe soest dat oanpakke?
Uh, no, ik ha dus, ik tink dat it by my echt wol komt omdat ik wat te folle yt gewoan en ek net echt altyd sûn, dus dêrom tink ik fan miskien is it wol goed om dat wat by te hâlden en dan wat, ja, kaloryen te tellen ofsa, dat. Ja.
En is dat yts dêr'tst fan seist, dat kin ik sels? Of soest dêr help of begeleiding by ha wolle?
No, ik tink dat ik it earst wol sels besykje wol, want dan kin ik ek miskien even sjen oft gewoan wat feroarings, want ja, ik wit sels ek wol dat it net echt sûn is wat ik soms allegear yt. En ik wit ek wat dan wol sûn iten is, ja, dat wit ik wol, tink ik wol goed. Uh, dus ik tink dat it earst wol miskien, dat ik even sjen kin mei, ja, wat lytse feroarings dan dogge en as dat net, net genôch helpt, dan kin ik miskien noch wol altyd help freegje.
Ja. Hé, en it is fan it voedingscentrum hast in app.

Ja, want dat ha ik dus heard, dat dat soms wol helpe kin.
Ja, en uh, wat tinkst wat in, foar in frou fan dyn leeftiid, in normaal oantal kaloryen op in dei is?
Ik ha wolris heard, ja, ûngefear twatûzen?
Ja. Ja, dus tusken de fyftjinhûndert en de twatûzen. Fyftjinhûndert is echt it minimum.

En twatûzen it maksimum. En witst, ast gewoan elke dei krekt op dy twatûzen sitst, dat is prima, mar kinst earst ek ris begjinne mei in oantal dagen gewoan ite watst no ytst en sjen fan hé, hoefolle krij ik binnen?
Dat is miskien ek wol goed, ja, want dan krij ik dêr ek wat, ja, wat in idee by.

Dus ik soe earst ris starte mei it gewoan byhâlden en dan sjochst ek metien fan yn welke maaltijden oft in hiel protte kaloryen sitte. Ik tink datst hjir en dêr skrikke silst fan dingen.
Ja, dat is miskien wol sa. Want ja, ik wit dus wol, ja, ik wit dus wol wat sûn en wat net sûn is, mar net echt fan dat ik wit hoefolle kaloryen alles, alles hat ensa. Dus dat.
Dus ik soe earst gewoan ris even in pear dagen sjen fan hé, hoefolle kaloryen krij ik no? Uh, en witst, miskien sitst wol elke dei al op trijetûzen. Ja, ast dan nei fiventweintichhûndert giest, dan boekst natuerlik al winst.

Ja, en dan soe ik it yn stapkes dwaan, hear. Want dan soe ik, ast bijvoorbeeld al op trijetûzen sitst, nei fiventweintichhûndert en dan nei twatûzen gean. Uh, ast sjochst nei in hiel protte diëten, dan sizze se fan no, frouwen kinne it ek wol rêde mei tûzen. Ja, yn myn beleving is dat echt te min, dus dat soe ik seker net dwaan.
Ik wurkje dus ek. En no ja, wat it ek is, as ik dan te min iten ha hân, omdat ik dan moarns ofsa net iten ha en dêrnei nei it wurk gean, dan ha ik dêr wol lêst fan. Dan wurd ik wol wat dûzelich ek en dan moat ik even wat ite.
No, en dan, faak as je op dat momint wat ite moatte, dan gripe we nei de ûnsûne dingen.
Ja, dêrom. Dêrom is dit, ja.
Ja, dus sa. Witst, dat dogge we allegear. Dus, doch ik ek. En uh, dus uh, it is goed om gewoan in fêst ritme dêryn te krijen, sadatst uh, gewoan de tiid hast om foar de sûnere produkten te kiezen. Uh, no, uh, as ik it sa hear, dan tink ik dat it in goed plan is. Mocht it no net wurkje en tinkst, ik wol der echt wat mei, uh, ik ha wol oare dingen noch om dy te ûndersteunen en te helpen. Dus kom dan foaral wer werom. Ik meitsje foar dy in ferwizing nei in podoterapeut.

No dat, ja dat.

Ik tocht dat dat júst noflik wie, dat ik gjin hakken draach. Mar kin ik dy soallen dan ek yn dy skuon dwaan? Of moat ik ek nije skuon?
No, ik tink dat se hjiryn kinne, mar ik tink dat skuon sis mar, dy't mei name by de hak wat mear ûndersteuning jouwe, dus wêr't dy hak wat steviger is, uh, dat dat better is foar dyn fuotten, want dan kipe se wat minder nei binnen.

En dan stean se wat rjochter.

Ja, en ja, witst, in gewoane sneaker, uh, in Sketcher, in Nike, dy hat eigentlik al in stevigere hak en dat soe tink ik al ferskil meitsje mei dizze skuon. Mar nim foaral de skuon dy'tst in protte draachst en mei name de skuon dy'tst yn it wurk oan hast, mei nei de podoterapeut, sadat dy mei dy sjen kinne, welke skuon binne wol en net geskikt foar steunsoallen.
Oké. En dat is wol goed?
Dus gewoan de tas mei skuon mei. En uh, datst mei de terapeut besjen kinst fan welke skuon uh, kin ik dan yn it wurk it bêste oan ha. Hé, en tinkst fan ik gean uh, uh, in jûntsje nei freonen ta en dit binne moaie skuon en dy wol ik graach oan ha, prima hear.
Ja, oké. Nee, want ik tink, ja, omdat ik ek benammen lêst ha by it wurkjen.
Juist. Dus dêr, yn it wurk is it belangryk datst de goede skuon oan hast en dat dy steunsoallen dêr goed yn passe.

Dus stim dat ôf mei de podoterapeut. Uh, no is it sa dat as minsken steunsoallen krije, we feroarje de posysje fan de foet, dus dat is in feroaring. Feroaringen dogge sear.
Oké. Oké, dat is ek wol goed om te witten, ja.

Oh, ja. En kin ik dêr noch wat oan dwaan? Want ik fyn dus, ja, ik fyn dus in wike thús sitten al.

Ja, dat snap ik. Uh, uh, nee. Pynstillers, dat is it iennichste dat helpt, mar it belangrykste is datst trochsetst en datst net tinkst, ik goai dy steunsoallen oan 'e kant, mar datst trochsetst.
Ja, want ik nim dus no parasetamol.

Mar kin ik ek in kear dan ibuprofen ofsa nimme? Want ja.
Seker, en ik soe in kombinaasje nimme. En dan meist trije kear deis twa parasetamol ha.

En trije kear deis ien ibuprofen, uh, fan fjouwerhûndert miligram. Kinst gewoan by de Kruidvat keapje. Uh, en do kinst sizze fan ik nim se tagelyk, mar kinst ek sizze, ik nim se om en om, dus ik nim moarns earst twa parasetamol en dan twa oeren letter nim ik bijvoorbeeld de ibuprofen en dan wer parasetamol en dan wer ibuprofen.
Oh, dat is miskien ek wol goed, ja.
Dan ferdielst it noch wat mear oer de, oer de dei.
Dêrom, ja. Ja, nee, dat kin ik dan wol dwaan, ja. Nee, want ik tocht altiten fan ja, dat wat sterkere spul, dat moatst mar net te folle nimme, mar ja.
Dat moat seker net te folle, mar goed, we moatte even in perioade oerbrugge.
Ja, en kin ik dat dan twa wiken lang gewoan dwaan?
Dat is gjin probleem.

Uh, hé, en, want ik snap, sjoch, witst, ik meitsje no de ferwizing nei de podoterapeut, mar ja, dêr sitst moarn helaas net, dat duorret even.

Ja, dy ha ik wol, mar dat is, eins binne dat fan dy, ja, fan dy sportskuon allinnich.

En oan de foet. Uh, en dan silst fernimme datst better rinst.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

Dat is hiel moai, ja, want dat is.

Dat is ek it wichtichste, wêrom't ik hjir no kom.
Ja. Dus dan krigest de ferwizing fan de podoterapeut mei dy mei, asjebleaft. Moatst sels even belje foar in ôfspraak. Uh, no, download de app fan it voedingscentrum.

En uh, sukses dermei en wol it net, en wolst der toch wat oan it gewicht dwaan, kom wer werom, want ik ha noch mear yn 'e kast.
Oké. Ja, tankewol.